Suster, ik ha lêst fan 'e kiel en dat ha ik wolris faker.
Ja, ik hear it.
Uh, no, dat witsto ek wol, mar ja, meastal giet it wol oer. Ja, de frou seit fan dat it komt fan it roken, ja, ik bin hjir no, ik bin no achtensantich en ik tink dat ik, mar ik begûn te wurkjen, en toen ha ik foar it earst al rookt. Dus ik, ja, ik rook myn hiele leven en eins soe ik no ek wol roke wolle, mar dat mei seker net hjir. Of uh?
Nee, dat, nee, hè, we meie hjir binnen net mear roke.

Nee, no ja, goed, ik ha it sa no en dan wol nedich, tink ik want ja, ik bin in bytsje wat nerveus oer, ja, wêr't ik no steeds lêst fan ha. Normaal giet it altyd wol oer nei in pear, pear wiken, mar ik ha no ek, ja, de kiel is wat rau, uh, wat, ja, wat in dikke kiel. As ik slik, no dan giet it net sa goed. En uh, ja, dan tinke je wolris op in gegeven momint fan ja, as ik al fyftich jier rook, ja, dat kin gewoan wol wat gefolgen ha. En uh, ja, ik kin der net fanôf hear, dus yn dy sin, ja, ik wit it is net goed, mar ik ha it gewoan nedich. Dus ja, ik kin, ja, ik bin no ek al sa âld, ik tink fan ja, it hat ek no gjin sin mear om op te holden, op te hâlden. Dus ik, ik smook gewoan troch. Mar goed, ja, ik ha no wol lêst en uh, no, lêsten toen, no, it wie fannacht noch, wie ik let op bêd en ja, ik krige, ja, fan de kiel gie it nei it ear ta. Ta. tink fan no, krij ik no earpine? En uh, no, dat hat in skoft, no, it kloppe wol aardich yn it ear. En uh, ja, dan gean je deroer tinken en dan krije jo pineholle en ja, it hat miskien allegear wol mei elkoar te meitsjen. Mar goed. jo tinke dan wol, wat soe it wêze? Wat ik sei, normaal dan giet it wol oer nei in pear wike, mar ja, it is no tink ik al, no, in wike of trije, fjouwer. Fjouwer. eins wurdt it allinnich mar erger.

Sekers.
En uh, dus jo tinke fan, no, wat is it? En ja, de frou dy wurdt ek wol ûnrêstich.

Dy sliept ek minder want ja, as ik dan de hiele nacht wat sit te hoastjen, dan witte jo wol hoe't dat wurket. En uh, dus ja.
Seit de, seit de frou ek fan no, no moatte jo mar stopje mei roken? Of?
No, dat hat se froeger wol faker sein. En uh, ik tink, sy wit wol fan hoe't it wurket by my en uh, ja, dus sûnder roken, ik ha wol in skoftke net rookt mar dêr waard ik ek net gesellich fan. Dus, en wat ik sei fan ja, ik ha no sa'n leeftiid, ik tink fan ja, it hat ek gjin doel mear om te stopjen, want ja, it is sa't it is.

Mar oan de oare kant bin ik wol in bytsje bang fan wat soe dit wêze.

En uh, fandêr dat ik eventsjes nei jo ta gean fan no, soe it net goed wêze dat ik even nei dokter ta moat. Want ja, it hâldt net op en ja, miskien is it ek wol gewoan in normale keelontsteking hear, want ja, as je roke, dan ha je miskien ek wat minder dat je, ja, wat in slechte wjerstân ha. Dus ik tink ik moat hjir mar ris even hinne. Ik ha hjir wolris even faker hjir op 'e gong hinne en wer rûn en ik tink sil ik it no dwaan, sil ik it net dwaan.

Mar ik bin no op it punt dat ik tink fan ik moat der mar even lâns, dat uh, ja.

No ja, myn hiele werkzame leven wol, want ja, yn dy tiid wie it ek normaal dat je roke, hè, want ja.

Der wie net ien dy't net rookte, dus dat
Nee, en úteinlik jo witte, ik wit, we witte allegear wol dat roke net goed is mar ik wurkje al lang yn 'e soarch. Uh, dus ik sil eigentlik noait tsjin in bewenner, hè, of tsjin de pasjinten sizze fan goh, stopje mar mei roken. Uh, hè, jo ha jo hiele leven rookt. Uh, jo geniete der eigentlik noch folop fan. Uh, hè, ûndanks dat der miskien wat oan 'e hân is, hè, jo jouwe no wat klachten oan, mar we witte úteinlik net iens oft it, uh, hè, mei it roken út te stean hat.
Nee, nee, nee, je tinke it omdat je ek op in gegeven momint hoastjen gean en dan tinke je fan oh ja, miskien, sjoch, ik hoastje wolris faker op syn tiid, want ja, as je swiere sjek nimme, dan witte jo dat je
Ik soe krekt sizze, dat neame we ek it rokershoestje.
No, sjoch, dat heart der ek by sis mar. Dus wat dat betreft. Mar goed, it is no, hè, lêst fan 'e kiel, dikke kiel, lêst fan it ear. No ja, wat min sliepe, frou sliept minder en dus ja. fan wat soe dit ris wêze kinne. Fandêr dat ik tink fan no, hè.

Ja, aspiryntsjes bedoele jo seker.

Mar dat helpt noch net folle?

Dat uh, sjoch, froeger wie it wolris fan, en dan sliepte ik faak better, hè, dan hie ik der wat minder lêst fan, fan 'e kiel. Mar uh, ja, ik, it is no tafallich, hè, it is de kiel, it hoastjen en it ear dus. Dan, ja, dan helpt sa'n, twa aspiryntsjes helje niks oan al dat
Ja, wat jo wolle, ja hear, ja.
En uh, ja, dy helpe net. It is net genôch. En ik bin wol benijd fan no, soe der wat, de frou sei ek wol fan no, miskien in hoastdrankje of wat oars. Mar goed, oan de oare kant tink ik ja, miskien is der wol wat mear oan 'e hân, dus.

Wat, wat moat ik no dwaan? Dat is eigentlik de konkrete fraach fan.
Kloppet. Uh, hè, mar ik ha toch noch.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

No, ik drink wol in soad kofje.
Wol in soad kofje.

Uh, dat is tot safier prima, mar úteinlik, it moat goed trochspiele, dus we advisearje sowieso ek altyd al, eigentlik as jo in bakje kofje nimme, nim der ek mar in glês wetter by.
Oké, want ik tink altiten fan focht is focht, dus oft dat no kofje is of wetter, dan helje ik leaver kofje, want dat fyn ik lekkerder dan wetter.
Ja, dat snap ik ek, mar uh, uh, ja, ik soe toch advisearje om der gewoan toch mear wetter by te drinken.

Want it docht gewoan sear, dus.
Dat is it soms it dûbelde derfan, it ja, it klinkt miskien nuver wat ik sis, mar úteinlik moatte jo dêr trochhine. It docht wol sear by it slokken.

Mar uh, hè, jo sille erfare troch earst mear te drinken, uh, dat der miskien al in kâns is dat jo miskien wol minder lêst fan 'e kiel krije. Of tuskentroch in ijsje, soe ek noch kinne.

Ja. No ja, ik.
Dêr soe ik earst wol mei begjinne.
Ja, ik tink altiten fan ik spui ek slym op, dat ik tink fan dat moat allegear derút. En ik bin bang, as ik dan wetter nim, dat alles nei binnen komt en dat ik dêrtroch miskien wol mear lêst fan krij, dat uh, mar dat is net sa.
Uh, nee, hè, no komme jo inderdaad ek mei in oar ferhaal dat jo eigentlik ek wat lêst fan slym hawwe.
Nee, ik hoastje dan, der komt, ja.
Der komme dus, der komt dus wol slijmvorming.
Der kaam altiten al wat út sis mar, mar tsjintwurdich wat mear.

En hat, hè, want jo, hè, nogmaals, gelokkich dat jo nei my ta kommen binne, uh, ha jo dat ek alris tsjin oare susters sein? Of dat dy sein hawwe fan goh, jo moatte alris der even yn foarsjen, hè? Hè, no ek, mei dy slimen en ferskillende kleuren.

En as se der wol binne, ja, se hawwe it wol gewoan hiel erch drok en dan wolle jo ek gjin ferhalen hâlde en sjoch, wat ik sei, ik hoastje altiten al. En ja, miskien is it no wat in oarse kleur, mar ja, oké, ik ja, ik hâld it net tsjin hun oan. Yn dy sin, ik tink dan altiten fan ja, dat is eins foar de dokter en no goed, dan moat ik hinne en dan doar ik net. Dus yn dy sin.
Nee. Mar, hè, ik bin wol bliid dat jo dit soart dingen no ek uh, oanjouwe, hè.

It binne no klachten fan pinekiel, mar dat jo toch ek lêst ha fan slijmvorming. Hè, en miskien hat it mei mekoar út te stean, miskien ek, ek net.

En it gie ek wat rjochting it ear.
Ja, it ear kloppet wat en it is krekt, ja, dat it hjir sis mar, hè, der sit hjir noch wat hurde bulten of ja, wat in ferhurding. Hè, sis mar ûnder de kaak. En dat uh, ja, dat dringt in bytsje nei it ear ta, dus dan tinke je al hé, der is of yts ûntstutsen of wat dan ek. Mar dat it der yts fanút de kiel sis mar dêrhinne giet. Dat is krekt ek, want ik lis dan op dat ear ek, dus miskien hat it ek wol dêrmei te meitsjen, dat it dêrhinne rint.
Dat, dat soe kinne. Hè, faak ha it iene en it oare wol mei mekoar út te stean natuerlik.

Ja, ik sil him even iependwaan. Dat, ja.

Uh, dus, en hè, jo jouwe eigentlik ek dúdlik oan, it spilet toch al in skoftke. En mei it iten, ha jo dan ek, hè, sis mar uh, hè, mei drinken, hè, jouwe jo erch dúdlik oan goh, dat is eigentlik wol wat ferfelend.

Mar hoe giet it mei it fleis iten? Uh.
No, dan is it ek wol, want dan fiel ik it wol wat troch de kiel gean.

De smaak is ek oars.
It is ek sa dat je tinke fan, uh, no, in oantal wike lyn wie it lekkerder as tsjintwurdich. En uh, je ha ek wat minder sin oan iten.
Ja, hè? Ja.
Dus uh, hè, ik merk ek wol dat it kwa, no, kwa enerzjy ek sis mar, no, dat ik minder enerzjy ha dan wol west is. Dat uh, hè, dus no ja, it spilet, mar it komt ek, ja, eigentlik, tink ik dan mar wer troch it minne sliepen. Hè, en ja, jo ha sliep al nedich.
It is faak in, in samenloop fan meardere dingen.

Natuerlik, ja.

Ja, dat is wol sa.
No, ik wit noch wol, froeger, froeger wiene wy op fakânsje en toen hie ik ek pine yn 'e kiel en toen wie ik by de dokter west en dy joech my in penisillinekuertsje.

En doe wie it samar oer.

Nee, dat, dat is ek sa, hè. Sa't ik no krekt yn, hè, yn jo kiel sis mar sjoen ha, is it bêst wol read.

Uh, hè, de parasetamol helpt úteinlik net. Uh, ik sil jo aanst de koarts ek noch even, hè, of even temperatuere.

Hè, dat moatte we ek net útslute.

Uh, hè, mei dy gegevens, no ja, hè, nim ik dat ek wer mei nei ús artsbesite. Ik wol hjir eigentlik net te lang mei wachtsje, want jo jouwe eigentlik wol oan fan goh, dit spilet al bêst wol in, wol in skoftke.

Uh, dus hè, hè, dus miskien dat jo toch wol in penisillinekuer, uh, krije. Uh, mar goed, dat sil de arts ek beslute, hè. Dus dizze dingen.
Dat heart, jout er net samar.
Dat jout er seker net.
Of as ik no sis fan ik ha hjir lêst fan, dan is it net sa fan uh.
Nee, hy sil, nee, hy jout dat net samar.

Want it is no moandei en hy kaam freeds tocht ik?
Hy kaam freeds, mar.
Mar moat ik dan wachtsje tot freed?
Uh, nee, yn prinsipe is der sis mar elke dei is der in arts, uh, yn hûs.

Uh, hè, ik ha noch in ferpleechkundige sis mar boven my. Dy giet eigentlik troch it hiele hûs. Uh, dus hè, dan is eigentlik myn taak om dizze ynformaasje te dielen mei de ferpleechkundige. En uh, miskien sjocht sy aanst sels ek noch by jo om it hoekje. Dat se tinkt fan no ja, it falt allegear by wize fan sprekken wol mei.

Hè, dan wurdt eigentlik alle ynformaasje fersameld. Uh, nei de arts ta en dêrnei wurdt der eigentlik in beslút nommen fan goh, we komme ek even, hè, of dat de arts ek even by jo komt.

Ik ha sels ek te lang wachte, mar ja, it wurdt no wol in bytsje beswierlik hoe't it no giet. Dus dat ik tink fan altyd noch dat penisillinekuertsje krije kin en it is oer twa dagen in stik better, no dat soe fantastysk wêze.
Ja. Hè, mar jo joegen ek, hè, fan it gie al wol eigentlik rjochting it ear. Ha jo faker ek lêst, no ja, fan it ear? Dat jo miskien ek minder hearre? Uh, hè, dat.
No, ja, sjoch, pine yn it ear hast noait eins.

Mar dat gie oer? Bijvoorbeeld, ha jo dêr no ek lêst fan, hè, uh, kin ek bêst dat it wat in
mei it hearren sis mar, of?

Ja, no ja, ik tink altiten fan in prop, dan soest wat minder hearre. En ik ha mear it gefoel fan dat it, ja, pine docht dêr. Dus yn dy sin, dan tink ik net oan in prop, dan tink ik mear oan in ontsteking dêr, dat uh.
Ja, júst.

Hè, dus yn dy sin, ja, it wie ek, ja, froeger hearde ik tink ik folle better dan tsjintwurdich, mar goed. It is net sa dat ik no tink fan ik hear niks mear. Ik ha hjir gjin apparaatsje achter it ear, dus yn dy sin.
Nee, mar dat hoecht ek net altyd.
Wat ik sei, fan no ja, it docht gewoan, ja, wat ik sei, fan it sit hjir ûnder de kaak, dêr sit wat, no, dy kant út, wêrfan je tinke fan hé, der is wat oan 'e hân eigentlik.

Hie ik al sein, fan de kiel derhinne.

Sekers, ja. Uh, no ja, ik tink dat we no in hiele hoop eigentlik bepraat ha, uh. Ik belje aanst de ferpleechkundige. Uh, en dan hearre jo fan my oft de arts straks uh, wol of net nei jo ta komt of hoe, hè, hoe't de lijn fierder is.
Ja, moai.

Kin it dêrmei sa?
Ja, ja, dat is goed.